Ik moat even lêze hear, wat it ek alwer is. Even sjen. Ja, no, ik tink dat ik hjir wol út kom. Ja.

Goeiemoarn.
Hoe kin ik jo helpe?
Ja, ik ha uh, sûnt in pear dagen, ik tink sûnt trije dagen, ik ha echt hiel bot lêst fan, ja, pinebúk. Under yn myn búk en ek oan 'e sydkant fan 'e búk. It docht my echt hiel erch sear. Uh, sa no en dan fiel ik hielendal neat mar dan op in gegeven momint komt der wer in pinegolf en dat, it is hast net út te stean.

Ja, ja. Ungefear trije dagen lyn.
En wie der noch in oanlieding foar dat it begûn is?
Uh, no, uh, ja, ik tink dat it in bytsje, ja, it begûn mei dy pinebúk. En toen hie ik op in gegeven momint ek wol yn 'e gaten, toen ik nei de wc gie, dat it, uh, ja, dat der ek wat bloed by kaam. Ik tink hé, dit is net goed, mar ik tink, ik wachtsje it even ôf. Mar ja, ik bin dy dagen dêrnei ek hieltyd bêst wol, ja, gewoan mislik west en ik ha ek in pear kear oerjûn en no, it wurdt eigentlik allinnich mar slimmer en dan mei dy pinebúk. Ja, ik fiel my gewoan helemaal net goed.
Nee. En dy pinebúk, dy spilet dus al trije dagen. Ik hear jo sizzen, ik jou der ek af en toe by oer.

Ja, en ûnder, ûnderyn ek.
En binne der noch dingen dy't dy pine erger meitsje of júst better?
Uh, ja, soms, as ik even lizzen gean, dan ja, ja, no ja, sels as ik dy pine ha, dan helpt dat sels net iens. Mar hè, faak dêrfoar of dêrnei, dan gean ik mar wer even lizzen want dan kin ik der even wat fan bykomme.

Mar eigentlik, as ik dy pine fiel, dan hat dat, hè, dan helpt dat net iens, dus dan kin ik eigentlik niks dwaan om it, ja.

Ja. Ja, dat slagget dan net, nee.

Nee, ik wit net wat ik mei mysels oan moat dan.
Ja. Nee, oké.
Sa sear docht it.
En uh, want jo seinen, ik ha oerjûn. Hoe, is dat konstant of is dat as jo echt sa'n pineflaach ha, dat jo dan oerjaan moatte?
Ja, eigentlik is dat it. Dus dan komt it tagelyk, dus. Ja, it is net de hiele tiid, mar ja, echt mei dy pine komt dat.
En it siet oan 'e sydkant fan jo búk seine jo, sit it dan mear links of rjochts?
Uh, mear links.
Mear links.

En ik hear jo sizzen dat foaral it pisjen, dat dat erch pynlik wie.

Ja, ik moat ek wol faker nei de wc, uh, ja, fierder, ja, it docht my dus sear en it hat dus, ja, der wie bloed by. Dus dat binne de dingen dy't my opfallen binne.

Ja, no, ik fielde my natuerlik hielendal net goed dus dat, no ja, ik ha gjin, ik ha it net opmetten, ik leau net dat ik echt koarts hân ha, mar ja, ik fielde my echt, ik fiel my noch steeds net goed eigentlik.
Ja. En hoe is jo ûntlêsting de ôfrûne dagen?

Net, gjin, jo ha gjin bloed sjoen by de ûntlêsting?
Nee, dat ha ik net sjoen, nee, nee.
Hielendal goed. En uh, hoe giet it foar de rest mei it iten en drinken?
Uh, no ja, ik moat altyd op myn iten en drinken lette, want ik ha ek diabetes, dus ja, dêr hâld ik altyd rekken mei en dat, no ja, dat giet op sich, ja, no dan ek wol reedlik uh, ja, no ja, neist dat ik my, no ja, gewoan net goed fiel as ik natuerlik sa'n pinebúk ha, dan ha ik ek gjin sin om te iten. Mar fierder probearje ik wol reedlik myn normale, ja.
Ja, mar mjitte jo sels de sûkers tuskentroch, of?
Ja, ja. Ja, dat hâld ik allegear sels by.
En jo sûkers binne wol stabyl de ôfrûne dagen?
Uh, ja, no, it ferskilt noch wolris, hear. Mar no ja, ik probearje it altyd wer sa gau mooglik wat op it gewenste nivo te krijen.

Nee, noait.

Nee, nee. Nee, dit is echt foar it earst.
En hiene jo sels al wat besocht tsjin de pine, ha jo parasetamol besocht tafallich?
Ja, parasetamol ha ik nommen en ja, ik tocht, ik gean mar ris yn bad sitten, in bytsje wat waarmte. Mar dat hat ek net echt in soad holpen. En ja, ik tocht dus, ik gean op bêd en dan miskien mei in krúk ofsa, mar nee, dat helpt eigentlik net.

Ik ha it net metten, nee, nee.
Nee. Hielendal goed. Dan soe ik jo noch wol even ûndersykje wolle, as jo dat goed fine. Meie jo wol even pleatsnimme op de ûndersyksbank en dan kom ik by jo.

Ja, ja.

En dan moatte jo even oanjaan oft it op in bepaald punt pynlik is.
Ja, hjir, dit is hiel pynlik.

Ja, links en rjochts, echt oan 'e sydkant.
Oké. Dan gean ik noch even, gean ik ek noch even drukken. En as dat ergens dan pynlik is.
Ja, ek hjir wer.
Ja, oké. En dan gean ik noch even, pak ik jo noch even beet.
Au, au. Dat docht echt sear.
Ja, presys. No, oké. Dan wit ik genôch. Dan tink ik uh, dat jo miskien wolris in nierstientsje ha kinne en dat dat wolris wêze kin wêr't jo lêst fan ha.

It soe ek noch wol kinne dat jo miskien in, ja, miskien toch yts fan in nierbekkenontsteking ha. Dat soe ek noch in mooglikheid wêze, mar oansjoen jo foar de rêst gjin koarts ha, tink ik net dat dat oan 'e oarder is, want foaral mei jo pine, dy't jo beskriuwe, mei dat jo sizze fan ik wurd hiel ûnrêstich fan 'e pine, ik ha net echt koarts, dan fermoed ik dat jo in lytse, in nierstien ha.
Oh, dat klinkt hiel slim, of dat it hiel slim is.

Wat kin ik dêroan dwaan? Want dat.
Ja, wat jo sjogge is dat eigentlik bêst wol in protte eigentlik dat wol krije, uh, en uh, wat we dêroan dwaan kinne is eigentlik net safolle, de measte minsken, dy sille dy stien toch echt sels kwyt wurde kinne. Meastal kin dat ek, uh, wat je wolris sjogge is dat it uh, dat dy stien eigentlik te grut is en dat dat passearjen fan dy stien troch de urinelieders, dat dat erch, dat dat bêst wol in protte pine jaan kin. Fandêr dat jo ek seinen fan hé, uh, ja, it pisjen docht my eigentlik it measte sear.

Dat is wierskynlik toch in stientsje dy't ergens dan noch dertrochhinne probearret te kommen.

Dat kin, dat kin dus wikselje, dat is mar krekt hoe snel oft jo dy stien eigentlik kwyt wurde. Uh, mar dat kin echt wol in oantal dagen oanhâlde, sa't jo no ek wol beskreaun ha. En uh, wat ik jo yn elk gefal foarskriuwe woe dêrfoar is dat jo fan my yn elk gefal op resept in dosearring ibuprofen krije. Dat is in wat sterkere pynstiller as de parasetamol. It is it bêste as jo dy dan twa kear deis nimme en dan ûnderdrukke jo foaral dy pynstilling.

En dêrneist soe ik jo ek noch wat oars foarskriuwe kinne, dat hjit tamsulosine. En dat kin derfoar soargje dat jo, ja, eigentlik jo urinebuis, dat dy wat wider wurdt en dat dy stien dus miskien wat makliker.
Ja, derút komt.
Uh, ja, dat dy der wat makliker trochhinne komt, ja.
Oké. En as dat dan, as dat dan safier is, ja, kin it dan ek wer weromkomme? Of kin ik yts dwaan om derfoar te soargjen dat ik it net wer krij? Want it is echt in freeslik gefoel.
Ja, no, wat je wol faak sjogge, is dat minsken dy't it oait hân ha, dy't oait earder nierstiennen hân ha, dat dy wol makliker it, ja, it eigentlik wer oanmeitsje. Uh, ik wit eigentlik net sa goed oft der ek bepaalde risikofaktoaren oan sitte, wêrop oft jo dat krije.
Ja, want ik smook bijvoorbeeld ek. Ja, ik tink dan fan hat it dêr ek mei te krijen? Ja, of it feit dat ik diabetes haw natuerlik. Ja, is dat dan ek, binne dat redenen dat ik dit sneller krij?
It smoken op sich net, uh, mar de diabetes, ja, dat soe der wolris ferbân mei hâlde kinne. Uh, dat soe wol, dat soe wol kinne.
Mar dat witte jo net seker?
Nee, dat doar ik jo sa ien, twa, trije net yn ien kear, yn ien kear te sizzen.
Nee. En, want ja, ik tink dan ek fan no ja, ek mei dat bloed, ja, soe it ek net in idee wêze as ik noch in bloedûndersyk krij? Want ja.

Is der net noch wat oars mis mei my, dat ik dit no krij?
Nee, no, wat we wol even dwaan kinne, is dat jo sizze fan hé, wy kontrolearje dy urine noch even. Dat woe ik eigentlik, dat is noch wol in goede om even te dwaan. Uh, en dan kinne we ek útslute oft jo net bijvoorbeeld noch in ynfeksje ha, dy't derby spilet. Uh, dus dat is noch wol in goed idee, mar in bloedûndersyk op sich hat net sa hiel folle mearwearde, dêr gean we eigentlik niks yn finen wat foar dat ûndersyk bydragend is.

Ja, eigentlik wol. Uh, mocht it no wol foarkomme dat jo, dat jo in oantal dagen sizze fan hé, de pine giet echt net of de oanfallen binne te heftich of ik wurd echt ûnrêstich, uh, of dat jo dus koarts krije en echt siik wurde, uh, nim dan even kontakt op, want dan ferwize wy jo troch nei it sikehûs, dan soe it wêze kinne dat de stien, ja, dat der toch in soart baktearje by kaam is, dat dy stien dus in ontsteking wurdt. Uh, en dan soene se yn it sikehûs in echo meitsje kinne. It soe ek kinne dat de stien dus, dat er dus net passearret en dat er dus te grut is. Uh, dan soene we him ek, dan soene we jo ek ferwize moatte nei it sikehûs om him dêr dan ofwol te fergrúzjen yn in soart aparte masine, of dat se him operatyf toch ferwiderje moatte.

Ja, oké. No ja, dat is net oars. It moat mar. Ik wit yn ieder gefal wat ik ha, dus bedankt dêrfoar.

Uh, nee, ik tink dat ik no genôch wit en ja, ik wachtsje it gewoan ôf.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

En sille we oars foar de sekerheid noch even in ôfspraak meitsje foar nije wike? Dat we nije wike yn elk gefal even kontrolearje kinne, ek hoe't jo urine derby stiet?
Ja, graach, ja.
En dat jo noch even delkomme kinne en dat we even sjogge fan hé, hoe stiet it derfoar mei de pine?

No, dan gean we dat, gean we dat noch even regeljen. As jo dan even nei de baly ta rinne, nei ien fan de assistintes, dan plant dy mei jo even in nije ôfspraak yn.

Goed, no, dogge we it op dy manier.